Uh, ik ha toch de ôfrûne fiif, seis dagen echt al hiel erch lêst fan 'e kiel. Echt tot in punt dat ik der eigentlik net fan sliepe kin, dat praten sear docht, dat iten sear docht. Uh, slikke docht sear. Ik ha al parasetamol naam, trachitol. Uh, nim it allegear mar op, mar it, ja, it helpt allegear net. It wurdt ek net echt minder, dus ik wit net echt wat ik no dwaan moat.

Ja, sayts.

Ja, fiif, seis dagen lyn.
En hast ek koarts of koarts hân?
Uh, nee, net dat ik wit, nee.
Nee, oké. En do seist, do hast al fan alles naam dertsjin?
Ja, ja. Dus gewoan de dingen dy'tst by de kruidvat ek keapje kinst, dus strepsil, trachitol, parasetamol.
Ja, ja. Oké, oké. En do bellest no, woest in ôfspraak by de húsarts, of wat wie dyn fraach fierder?
Ja, ik soe graach witte wolle wat, ja, oft it, oft dit wat erchs is of dat ik der wat tsjin dwaan kin, want ik merk dat ik der gewoan net hiel goed ûnder bin. Ik ha der bêst wol hiel folle lêst fan.
Oké. Ja, yn prinsipe is it sa dat, hè, pinekiel kin natuerlik feroarsake wurde troch in firus of troch in baktearje. Uh, ja, it is eigentlik, ast gjin koarts hast, is it eigentlik toch in kwestje fan ôfwachtsjen. Uh, hoe giet it mei it slikken, lukt dat noch wol, kinst noch wol dyn speeksel trochslikke?
It lukt wol, mar it is net aangenaam.
Mar it is pynlik.
Dat is net, net lekker.
Nee, no, ik hear, do bist wol in bytsje heas mar do kinst wol gewoan noch prate ek. Kinst de mûle goed iepenje?
Ja, dat op sich wol. Dêr ha ik gjin lêst fan.
Oké. En do kinst dyn speeksel dus wol goed trochslikke ek. Oké, no, dat is wol belangryk. Uh, wat wy altyd advisearje, is dan toch om inderdaad parasetamol te nimmen, om in spegel dêrfan op te bouwen, dus fjouwer kear deis twa fan fiifhûndert nimme. Uh, dat gewoan even standert dwaan. Want it is hiel belangryk om júst in hiel protte te slikken, want elke kear asto slikst, dan reinigesto de kiel en dêrmei helpst it lichem om ja, dy kielûntstekking te oerwinnen. Mocht it no sa wêze datsto koarts krijst, uh, datsto in dikke swolling bijvoorbeeld oan ien kant fan 'e kiel krijst of datst de mûle net mear iepenje kinst en it speeksel net mear trochslikke kinst, ja, dan moatst sawiesa wer belje. Uh, en oars is it echt in kwestje fan ôfwachtsje, en dat kin inderdaad soms bêst wol in tiidsje duorje. Hè, soms kin dat bêst wol in wike as twa bijvoorbeeld duorje. Mar it moat net sa wêze dat de klachten slimmer wurde wer fanôf no, it moat no steeds in bytsje better wurde eigentlik.

Ja, want ik ha der no al wol fiif dagen lêst fan.
Ja, ja. No, ik kin my foarstelle dat dat lang fielt en dat dat hiel ferfelend is, mar goed, it lichem hat gewoan langere tiid nedich om dat op te pakken en om dat, ja, te bestriden.
Dus, dus fierder wurdt it gewoan ôfwachtsje en parasetamol slikke.
Ja. Mochten de klachten slimmer wurde, dus do krijst koarts, uh, of in swolling yn 'e kiel, foaral oan ien kant bijvoorbeeld, uh, en de klachten dus echt slimmer wurde, dan eefkes wer belje.

Parasetamol nimme.
Ja, mar fierder gjin?
Brûkst oare medikaasje ek noch of net?

Ja, mar dan wol trochgean mei de parasetamol, eventueel foar de nacht bijvoorbeeld in ibuprofen derby. En as it better giet, dan stopst earst wer mei dy ibuprofen en dan letter eventueel mei de parasetamol wer.
En kin ik dat ek kombinearje mei sliepmiddelen bijvoorbeeld?
Dat soe ik net dwaan, nee. Dat soe ik echt net dwaan, nee, nee. Nee, gewoan echt, hè, ast dy pine goed bestride kinst, dan sil it sliepen nei ferwachting ek wer better gean.

Hè, as dat de reden is yn ieder gefal datst net sliepe kinst.

No, it kinne ek oare redenen wêze natuerlik, mar sa't it no de keelpijn sa, kielpine, ja, ja. Ja?

No, goed, dan dogge we dat.